No, hoi.

No, uh, ik ha lêst fan myn foet. Foaral it ûnderste gedeelte fan myn linkerfoet. Uh, ja, ik ha it, ja, ik wit net hoe lang no, in pear moannen tink ik. Uh, ha ik dit probleem hân. Uh, ik ha it foaral as ik echt te kuierjen gean of as ik foar langere tiid yts doch, mar ik ha it ek as ik te lang stilsit, dat ik der lêst fan ha. En ja, ik ha ek in kantoarbaan, dus ik sit hiel faak gewoan foar langere tiden en ja, nei in pear oeren dan krij ik der wer ek lêst fan, dus it hat ek effekt hân op myn wurk en beweegjen yn it algemien. Uh, ja, it wurdt slimmer merk ik. Dêrom bin ik hjir no.

En wêr sit it? Want je sizze de foet, sit it by de teannen? Of sit it bovenop? Of sit it ûnderop 'e foet?

Uh, dus de achterkant. Ja, de ûnderste, achter, dat gedeelte.
Miskien kinne we better even sjen inderdaad fan wêr, dat je it my ek even oanwize. Meie de skuon wol even út en de sokken even út, dan kin ik it even besjen. Dan meie je wol even oanwize wêr't je presys lêst ha.
Ja, it is dit stikje hjir As ik it no sa yndruk, dan fiel ik it net echt, mar it is foaral as ik echt.
By it rinnen.

Ja. It sit echt ûnder it hielbot sjoch ik wol. Uh, ja, it liket my, dit kin wolris inderdaad in hielspoar wêze. Uh, ha je, binne je dêr bekend mei? Ha je der wolris fan heard?
Ik tink, ja, in bytsje? Ik wit net sa goed wat it is, mar ik ha der wolris oait fan heard, ja.
Oh ja. Ik sjoch yn ieder gefal gjin ontstekingen of wat dan ek, hè, it is net read, it is net waarm of wat dan ek. Hè, dus wat dat betreft kinne we dat útslute en omdat je wol spesifyk dat plak oanjouwe dêr echt ûnder it hielbot, hè, dêr sit as it ware it oanhechtingsbot tusken pezen en it hielbot. Hielbot. dat, ja, dat is wol hiel kenmerkend foar, hè, foar hielspoar. Dus je meie de skuon wol, de sokken en de skuon wol even wer oandwaan. Dy oare foet hiene je gjin lêst fan, hè? It wie ien foet.

No, dan sil ik, dan meie je de skuon en de sokken wol even wer oandwaan. Dan sil ik jo sa noch even wat ynformaasje meijaan. Uh, ja, hielspoar dat is uh, hè, dat is inderdaad kenmerkend foar wat je sizze fan as je lang steane, rinne of moarns as je de earste stappen sette, is it faak it pynlikst. As je rinnen gean, neidat je faak sitten ha en oan it begjin fan in sporttraining. Hè, dat wiene eigentlik de dingen dy't je ek herkenden, hè? Ja, uh, no ja, it is net hielendal dúdlik wêrtroch hielspoar ûntstiet. Mar wat der eigentlik wol mei te krijen hat en ja, dat is toch wol it oergewicht dat je ek ha. Uh, dus it liket my ek sawiesa ferstannich om dêr wat oan te dwaan. Ik wit net, binne je dêr ek al wol mei beuzich?
Ja, nee, it fluktuearret eigentlik fyn ik, ik tink foaral de lêste tiid, no't ik in kantoarbaan ha, dat ik wat minder beweech, dat hat wol ympakt hân en faak nei wurk, dan bin ik ek wurch en dan ha ik gjin nocht om yts te dwaan. En ik merk, ja, dat, ik merk gewoan yn 'e simmertiid, as ik fakânsje ha, dan fal ik wol wat ôf. Uh, dus ja. Mar miskien moat ik dêr wol wat mear fokus of prioriteit oan jaan, omdat ik, ja.
Sporte je fierder ek? Of?
Uh, froeger wol mar de lêste pear jier net echt, ik hie faak, ik wie grut fan fan swimme, mar ik kin der no net echt tiid foar fine. Uh, mar ja, miskien moat ik dat gewoan, ja.
Ja, it liket my wol ferstannich, hè, want yn kombinaasje, hè, it overgewicht yn kombinaasje mei it sittende wurk, dat we ja, is eigentlik funest wat betreft de hielspoar. It is júst belangryk om wol yn beweging, ek wer net te folle, dus gean no net ynienen sporten, wat je earst net dogge, en dan ynienen hiel yntinsyf, want yn 'e sport moatte je ek opbouwe, teminsten mei hielspoar. It is faak in langduerige kwestje, dus it is ek net dat ik sizze kin fan no, twa, trije maand is it klear. Uh, wat soms wol helpe kin, is as je soaltsjes krije, omdat dat soms even wat nofliker fielt. Mar probearje wol wat mear yn beweging, want dat lange sitten en dan wer yn beweging is eigentlik net goed. Uh, en probearje, sa't je seine, je swimme wol, dat is eigentlik júst in hiel goed ding. Dus probearje dat yn ieder gefal wer op te pakken, sa't je ek wer wat oan it oergewicht dwaan kinne. Uh, seker is dat ek goed foar de hielspoar wol, want dêr belêste je it fierders ek net mei.

Dus uh. Uh, en as je echt in hiel protte pine ha, dan kinne je eventueel parasetamol nimme. Mar ik wit net, nimme je dat no ek al wol?
Ja, ik ha dat, dat doch ik no wol, as ik der lêst fan ha, mar ik merk dat it net echt genôch is. Uh, it helpt wol in lyts bytsje, mar uh, ja, faak net. Dus ik frege my wol ôf, miskien is der yts fan pynstilling dat ik brûke kin, as ik echt dy mominten, dat it hiel slim is? Dat ik in hiel folle, ja, in protte pine ha?
Ja, snap ik hear. It bêste wat je eigentlik dwaan kinne, is ja, op it momint dat it hiel heftich is, hè, ja, je sizze fan it komt en it giet, mar op de dagen dat it hiel heftich is, dan soe ik wol gewoan parasetamol advisearje, want ek al sizze je fan, dat docht noch eigentlik net folle, mar it hat pas mear wurking as je wat in, ja, in spegel opbouwe, hè. Dus as je sizze fan no ja, ik nim sa no en dan in parasetamol, dat helpt mar krekt eefkes, hè, dan is it in oerke en dan is de wurking eigentlik wer foarby. Mar as je echt witte fan no ja, in pear dagen, ik ha echt goed lêst, nim dan wol kontinu. hè, dus fjouwer kear deis twa parasetamol, dan bouwe je wat in spegel op en dan helpt it eigentlik ek wat langer.

En dan is it ek wat gedurende de deis dat je der wat oan ha. Hè, probearje dat ek gewoan wer ôf te bouwen op it momint dat je sizze fan no, it giet gewoan folle better wer. Uh.
Is it ek in idee om ibuprofen te nimmen? Dat ik gewoan wat mear, wat ekstra, ja, derby haw?
Ja, it wurdt wolris dien, mar ja, it soe net myn advys wêze. Want parasetamol soe eigentlik yn prinsipe genôch wêze, en ibuprofen dat kin ek wer oare bywurkingen ha, hè. Dan kinne je wer lêst fan 'e mage krije, lêst fan 'e darmen, uh, dat hat net de voorkeur. As je sizze fan hè, ik krij it net allinnich mei parasetamol, dan soene je eventueel ek noch wol diclofenac gel, hè, voltaren gel, kinne je der eventueel noch op smarre.

Dat wurket mear lokaal en dat hoecht net, hè, dat hoecht net oraal ynnommen te wurden dus dat hoecht net troch de rêst fan it lichem. Dus eigentlik allinnich op dat plak wêr't je ek lêst ha.

Dus dan soe ik leaver dat advisearje dan de ibuprofen.
Oké, goed om te witten, yes.
Uh, der binne noch wol wat oefeningen wat je sels ek noch dwaan kinne. Uh, dy oefeningen dy stean allegear op thuisarts.nl, dus ik sil je noch even in link dêrfoar stjoere. Hâld it even in bytsje yn 'e gaten, hè, as je sizze fan de pine wurdt eigentlik allinnich mar erger yn pleats fan better, uh, it wurdt read, dik of waarm, hè, dan kinne dat toch wol wat tekenen fan ontstekingen wêze, dan moatte we toch mar graach wer sjen. Uh, ja. Foar de rest, it is net begûn neidat je fallen binne? Of in ûngelok hân hawwe ofsa, hè?
Uh, nee. Ik moat even tinke. Mar ja, neffens my is it gewoan in kear begûn, ik wit net oft der yts spesifyks, ja, ik tink, net dat ik herinnerje kin.
Nee, oké. No ja, ik uh. Witte je sa earst genôch, wat betreft de hielspoar?
Uh, wat seidest? Ik wie even fuort.
No, ha je fierders noch fragen? Of is dit earst foldoende?
Uh, neffens my wie dat alles. Ja, want ik hie, ik tocht miskien dat der yts, dat de pees dan ûntstutsen wie ofsa. Mar neffens my is dat net, net, dat wie in idee, dat ik hie it even opsocht, ik wit dat googleje net altyd handich is, mar dat ha ik even dien. Dat wie in fraach fan my, mar miskien is dat net.
Uh, it is net sa sear ontstoken, mar de pees, ja, der is waarskijnlik te lang te folle spanning west op dy pees, en uh, ja, dat lûkt dan hiel hurd oan dat plak, hè, wêr't se fêstsitte oan de hiel. En dat soarget eigentlik foar de pine. Dus net sa sear fanwegen de ontsteking, mar sa't ik sei, dit is wol in langdurend yts. Ik jou je noch wol even in ferwizing mei foar soaltsjes, dan kinne je sels sjen oft je dat wolle of net. Uh, mar in podoterapeut kin dêr even yn meisjen. En ja, ik ried toch wol oan om mei dat oergewicht oan 'e gong. Dus as je sizze fan ja, dêr wol ik ek wol graach wat mear oer witte, dan kin ik jo dêr ek noch wol wat oer fertelle. Fan, uh, kwa?

Dat stiet foar gecombineerde leefstijl interventie. Dat is wat de diëtisten hjir yn it doarp ek dogge. Dêr kin ik jo foar trochferwize. dat is eigentlik in diëtist dy't samen mei jo sjocht fan no ja, wêr komt it oergewicht wei, is it in kombinaasje fan te weinich sporten, is it it. Uh, en dy sjocht dus eigentlik net allinnich, hè, it is net in diëtiste dy't allinnich nei it iten sjocht. Dy sjocht eigentlik nei it hiele plaatsje. hè, de hiele leefstyl. en. En se giet dus echt mei jo oan 'e slach wat betreft de leefstyl, dus net allinnich it iten. Want dêr leit net altyd de oarsaak yn. Yn. it is echt fan wat dogge je daagliks, uh. Uh, wêr kinne we wat oan dwaan. Se kinne jo ek begelied sporte, is ek wat se dwaan kinne. En ik sjoch yn jo dossier, jo ha ek alris in kear earder frege nei spuiten foar it.

It is ek sa, as je in jier lang dat programma folge ha, en it hat te weinich effekt, hè, je falle te weinich ôf of it docht eigentlik hielendal niks, dan komme je ek foar fergoeding yn oanmerking.
Oh sa, oké.
En dan soene we eventueel dêrop oergean kinne, dy spuiten, want in maagverkleining seagen jo net sitten, lês ik wol. Hè, sjirurgyske yngrepen binne dan inderdaad wol wat, ja, dat snap ik, dat dat te folle is. Mar dat soe miskien noch in idee wêze, dat se samen mei jo sjocht fan ja, hè, dat it net allinnich in dieet is, mar dat it in oanpassing fan de leefstyl wurdt.

Dus dan kin ik jo dêr ek noch even foar trochferwize, as je wolle?

Oké, perfekt. Dankjewol.